Goeiedei.
Goeiedei.
Ik rin in bytsje krom en ik bin by de húsdokter west en sy hat sein dat ik diabetes twa ha. Ik bin ek al âld, ik wit net sa goed mear hoe't alles sit en wat it is, mar se sei dat ik nei jo ta koe, dus hjir bin ik.
Foar de fuotten. Oké. No, gean mar even sitten. En hoe âld wiene je, seine je?
Ik bin fivensechstich jier âld.

No, ik moat ik hiel faak pisje, yn 'e nacht, oerdeis, ha in hiel soad toarst. Ja, ik bin eins altyd wol wurch. Uh, en ik bin ek in pear kilo's kwytrekke.
Oké. No, om even nei jo fuotten te sjen, dy sjogge der op sich noch wol goed út, mar it is altyd wol hiel goed, sowieso foar iderien, om je fuotten goed neisjen te litten. Want binne je al by de húsarts west?

Ja, hy hat sein dat ik sûkersykte ha, en dat ik dêrom lêst fan myn fuotten ha en dat ik my hiel wurch fiel en, ja, hy hat sein dat ik nei jo ta kin om faaks de pine te ferminderjen en om te sjen nei myn fuotten. Hoe't it sit.
Ja, goed, dan sille we earst even in apparaatsje pakke, kinne we even sjen oft je noch genôch gefoel yn 'e fuotten ha. En dat dogge we even mei in stimfoarke, dy brûkt in pianoman ek, om syn piano te stimmen en sa dogge wy dat ek even by jo op 'e foet. We sette him op 'e achterkant en dan tikje we him even oan. En dan sette we him op jo foet. En fiele jo dan wat?
Ik fiel noch neat.

Nee, ik fiel noch neat.
Op 'e oare foet ek net, dus. Oké, en dan ha we noch in apparaatsje, dat hjit in monofilament, dat dogge we dan ûnder de foet even, en dan moatte je de eagen even tichtdwaan en dan fiel ik even hjir en dêr. Fiele jo al wat?

Dêr in bytsje en dêr in bytsje? Oké. Dan wit ik yn alle gefallen dat ik hiel foarsichtich wêze moat mei it neilknippen en it ieltsnijen oan jo fuotten. En dan kin de behanneling wol trochgean. En ik wit net hoe't jo fersekere binne, mar je kinne ek ris even by je soarchfersekering sjen ynformearre, oft je der ek foar fersekere binne. Want dan kinne jo in fergoeding krije, foar myn wurk. En wiene der fierder ek noch fragen?
Ja, want ha ik ek rare plakken oan myn fuotten?
Nee, se sjogge der yn prinsipe wol goed út, mar je moatte der goed om tinke dat je nei it dûsen of fuotsjebaden goed de fuotten ôfdrûgje en foaral tusken de teannen moat it goed drûch wêze, want oars krije je gau iepen plakjes.
Ik kin sels net mear sa goed bukke en der is net altyd ien dy't my ôfdrûgje kin.
Nee, dan soene je de foet op 'e handoek sette kinne en dan sa foarsichtjes tusken, ik wit net oft je ek bern ha of dat je ek âlde ruften ha, dat wol ek wol helpe, dy binne hiel sacht, en dan kinne je derop stean gean en dan sa tusken de teannen drûgje hinne en wer, en dan kinne je it ek drûch meitsje.
En ik ha dus diabetes twa.
Dat tink ik al, dat de dokter dat sein hat. Type twa. En ha je ek medisinen krigen?
Ja, mar ik wit net mear hoe't dy medisinen hjitte.

Dat soe kinne, dus dan krije je in piltsje deis.

En binne je ek nei de diabetesferpleechkundige west? Om it yn kaart te bringen, hoe't jo sûkers binne?
Ja, sy hâldt it by.
Ja, mar je hoege dus noch gjin ynsuline te spuitsjen?
Nee, noch net. Mar wannear soe dat wol moatte?
Ja, dat witte je net. As je goed derom tinke dat je genôch bewege en goed je leefstyl oanpasse, dan kinne je dat noch in hiel lang skoft keare.
En wat is dan diabetes ien?
Type diabetes ien komt eigentlik mear by jonge minsken foar, ûnder de tritich jier, en ek wol by bern, en dan werkt de hiele alfleisklier, de eilandjes van Langerhans, dy werke dan helemaal net, dy ha in aangeboren afwijking.
Myn dochter dy hat sels ek in bern krigen, myn bernsbern. Soe it kinne dat trochdat ik diabetes twa ha, dat sy dan diabetes ien krije kin?
Nee, dat hat niks mei mekoar te meitsjen.
En diabetes twa kin se ek net troch my krije?
Diabetes twa dat neamden se froeger in âlderdomssykte. Dat komt meastal troch overgewicht, hè, dat je wat oergewicht ha, dat je te swier binne en te min bewege. En oanleg, ek. Hè, dêr sit dus wol in erflike faktor yn.
Ja. Dus. En foar hoe lang jildt dy erflike faktor, jildt dy foar altyd? Of inkeld wannear't dyn pake en beppe of heit en mem diabetes hat?

Hoe fierder oft dat fuort is, hoe minder kâns oft je ha. Hè, it is net sa fan, it kin wolris in geslacht oerslaan hear, dat sil wol, mar dan ha je wol wer minder kâns. Mar as je fierder sûn leve, dat is noch folle belangriker as dy faktor.

No, dat is hiel seldsum. Dat is fansels omdat je fuotten it fierste fan je hert ôf sitte, hè, fan je lichem ôf sitte, stjerre dy senuwkes dus it earste ôf en dyn bloedtoevoer. Dus dêrtroch kinne dy wûntsjes ek slechter genêze. En ja, dan kin dat yn in hiel ekstreem gefal liede tot amputaasje, mar dat besykje we sa folle mooglik tsjin te gean. En dêrom is it sa belangryk dat je dus by in diabetesferpleechkundige komme, dy't jo om 'e safolle wiken sjocht en by in pedikuere, dy't jo fuotten goed yn 'e gaten hâldt, dan kinne je hiel bêst, hiel bêst, dermei leve.

As je goede sokken oandogge, hè, it leafst naadleas, en oars kinne je as je hoazzen drage, panty's drage, dy kinne je omdraaie, sadat de naden oan 'e bûtenkant komme, dan ha je minder kâns op wûntsjes. En je moatte, wat ek in hiel goede ried is, alle dagen foardat je moarns de skuon oandogge, leaver net te folle op bleate fuotten rinne, eigentlik leaver helemaal. Dus besykje dat te foarkommen, omdat je miskien wat minder gefoel yn 'e fuotten ha as in normaal minske. En dan ek moarns de skuon even fiele mei je hannen, sit der ek in stientsje yn of even op 'e kop hâlde, rûgelje it derút. want it minste of geringste kerltsje yn 'e skoech kin in wûntsje feroarsaakje.
Kin ik ek pleisters op myn wûntsjes dwaan? Of?
Leafst, toch wol, as je in wûntsje ha, dan kinne je it bêste dêr in luchttrochlittend pleisterke op dwaan. En net plastic pleisters.
En ha jo noch oare advizen foar my?
Goede, stevige skuon drage. Dus net te folle op 'e foarfoet rinne, mar even nei de punthakken, dat soe ik net mear dwaan, en no ja, sa't ik sei, net mear op 'e bleate fuotten rinne en der binne tsjintwurdich ek goede skuonwinkels mei ortopedyske skuon, hè, dat binne gjin oangepaste skuon, mar dêr sit wol in ortopedysk foetbêd yn, spesjaal foar diabeten. Dy skuon binne wol wat djoerder, mar dan ha je ek wat.
Ik wenje dus yn in ferpleechhûs, mar moat ik ek myn ferpleechsters yts spesifyks oanjaan dat sy foar my dwaan moatte? Of yn 'e gaten hâlde moatte?
No, je kinne der yn elk gefal even om tinke as se jo fuotten waskje, dat se it goed ôfspiele, dus goed de sjippe fuortspiele, dat der gjin sjipperêsten achterbliuwe, en goed tusken de teannen ôfdrûgje.
Oké, tankewol.